Goeiemiddei menear, ik ha trochkrigen fan de spoed dat jo uh, hyt wetter oer de hân, sean wetter oer de hân krigen ha.
Kloppet. Ja, ik wie wetter oan it sieden en ja, doe vloog dy kanne út 'e hand en allegear wetter oer de hân hinne. Dus ja, dy is no ferbrând.
Dat is hiel naar om te hearren. En dêrnei, wat jo doe dien ha, dat is goed kuolle. Goed ûnder de kâlde kraan holden.

No, it docht wol pine inderdaad.
En der sit wol ferbân omhinne.
Ja, dus ja, ik wit net oft dat goed is om it ferbân deromhinne te dwaan, uh, mar ja.
It is, in brânwûn bedekke is altyd in goed plan, want do kinst uh, der aardich wat hjitte fanút ferlieze en ek noch wat focht út ferlieze en ek kin it makliker ynfektearje, omdat dyn hûd, dat beskadigde barriêre nei de bûtenwrâld ta. En uh, dy is dan beskeadige, dus dan kinst ek makliker ynfeksjes krije. Dus it is sawiesa goed, mar we sille sawiesa wol it ferbân derôf helje moatte. Moatte we wol even nei sjen fan hoe, hoe slim de saak is. want uh, neidat jo it yn it ferbân dien ha, sieten der ek blierren op?
Uh, der wie, wie wol in stikje, ha ik net nei sjoen, mar it wie wol in bytsje wyt oan 'e boppekant, uh, dat like wol op in blier inderdaad. Dus uh ja, dat uh, ja.
rinne litte, net kapot lûke, net kapot prikke, gewoan litte. Dat is faaks it bêste.
Ja, ik tocht fan no ja, miskien moat der ek noch wol wat fan salve of wit ik folle wat, mar ja ik ha der ek net fierders

Dus uh, toen bin ik daliks hjir mar hinne kommen.

Ja. Ja, ik ha mar even wat parasetamol ynnaam, want ik hie toch wol in protte pine.
Ja, ja, dat is sawiesa in goed yts, om even tsjin de pine even parasetamol te nimmen. Uh, even sjen.
No ja, miskien moatte jo earst even sjen wat der oan 'e hân is, wat der ûnder it ferbân sit.
Ik sjoch wol dat der blierren op sitte, dat is wol dat, is it faak wol wat slimmer ferbaarnd west, mar dy sille net uh, deselde ja, bliuwende klachten oerlitte as by oare minsken dy't bijvoorbeeld ek sean wetter oer harren hinne krigen ha. Wat sa lang, yn prinsipe by brânwûnen, sa lang it noch sear docht, is it eigentlik wol, is it eigentlik wol in goed teken. Dat klinkt hiel frjemd om dat te sizzen, as it sear docht is it goed, mar as it wat fierder ferbaarnd is, en jo kinne de pine net mear fiele.
Dan binne de senuwen fuort.
Dan binne de senuwen inderdaad fuort.
Ja. Ja, oké. Dus dat is posityf nijs, posityf nijs yn elts gefal. Ja.

Ik brûk, brûk myn hannen de hiele dei, dus ja.

Dan is it wat oars, ja.
Komt it oars Ja, jo kinne noch wol trochgean mei klusse, mar ja, it sil wol sear dwaan as jo ergens by lâns skave of uh, der yts op krije. En dat is yts wat gewoan even de tiid nedich hat om wer uh, om wer te helen.
Ja. Nee, ik kin miskien wat lêst krije, de wanten oan, dus uh, miskien, it kin wat helpe, mar miskien ek net.
Ik soe wol advisearje, as jo wanten oan dogge, snel even earst wat oars oer de hân hinne te dwaan. Want by brânwûnen is it advys foarnaamlik losjes farskhâldfoalje deromhinne dwaan, dat trochsichtige plastic. Watst ek oer de panne hinne dochst as it even yn 'e kuolkast moat en dat in bytsje losjes deromhinne te dwaan, want it soarget derfoar dat it goed fochtich bliuwt en dat it focht op 'e hannen bliuwt en dat der sa min mooglik oarsaken by komme kinne en jo moatte faaks wol wanten oan ha, ik soe dat wol dwaan, mar ik moat wol sizze, dat sil net lekker wêze om dy wanten oan en út te dwaan.
Nee, nee. Oké. Nee. En uh, en as ik dat plastic deromhinne doch, uh, moat ik dat in pear kear per dei even ferfarskje? Is dat it bêste? Of?
Gewoan in pear kear per dei ferfarskje.
Ja, want it binne nochal stoffige omjouwingen wêr't ik wurkje.
En goed, sa gewoan goed skjinhâlde, skjinhâlde, skjinhâlde, ôfspiele. Net mei jo, gjin djoer guod deroerhinne smite of ûntsmettingsalkohol, uh, dat sil brâne en brâne en it sil net lekker wêze. En dat makket ek uh, de wûn in bytsje dea om it sa mar te sizzen. It makket, it hâldt, de ontsmetting, it is alkohol, dat makket de boel dea. En dat makket gjin ûnderskied tusken uh, nuvere baktearjen en dyn eigen lichem dy't de boel oan it regulearjen is.
Nee, nee.
Gewoan lij wetter, ôfspiele en drûch deppe en fanút dêr fierder gean en wachtsje totdat it wer heelt. En oer it algemien, brânwûnen mei blierren, dy't net treddegraads binne, is it faak in, is it faak maksimaal twa wiken wannear't it wer better is.

En even sjen. Medisinen tsjin de pine, want ja, is myn advys parasetamol. Meist trijetûzen milligram per dei ha, dus twa kear fiifhûndert. En as it dan noch steeds net goed is, ibuprofen bynimme. En as it dêrnei noch steeds echt sear docht, kinne we wol sjen nei salve mei lidocaïne deryn, sadat it lokaal in bytsje ferdôve is.
Oké. Ja, no. Hoopje dat ik dêr yn alle gefallen sûnder kin, sûnder kin de kommende tiid. Tinkst ek dat der in lidteken oerbliuwt?
Uh, oer it algemien, wannear der, wannear no ja, de senuwen net oantaast binne, dus it net hiel djip is, giet it mear, giet it meastal wol sûnder lidteken oer.
Ja. Oké.

Ja. En uh, ik moat der net oan pûlkje tink ik?
Nee. Gewoan wetter. As der in blier sit, lekker sitte litte, as dy barst, goed ôfspiele, goed skjin hâlde en sa min mooglik deroan pûlkje. It lichem sil sels de boel reparearje en uh, hûd dy't stikken is fuortwurkje.

Nee, ik leau it net. Ik tink dat dyn ferhaal wol, wol dúdlik is.
Bêst genôch. As der wat is uh, harkje oan de
Ja, nee, wis, as ik mear pine krij of wat ek mar, dan uh.
As it wol uh, nei de tiid wol hiel erch read wurdt, of uh, of je fertrouwe it net of der komt wat uh, pus mei. Graach weromkomme, want dan kinne we der wat tsjin dwaan. Dan moatte we miskien mei antybioatika gean wurkje omdat der miskien in skimmelynfeksje is. Mar salang't dat der net is, gewoan trochgean en uh, ja. Sûnder hân by it wurk uh, faaks mar eventsjes mei links slaan

It sil wat dreger wurde.